Ja, ik kom foar myn soantsje hjir. No, dy ha ik mei, mar der is yts net goed.

We tinke dat er miskien wetterpokken hat, want hy hat wol plakjes, mar dêrneist ek, de wetterpokken, dy ha wy ek allebei wol hân.

Mar uh, no, it fielt net goed, dus we binne hjir even hinne kaam, ja.
Want hoe lang hat hy dy plakjes al?

Sa't wy it sels ek wol hân ha, mar uh.

No, ik merk dat er hieltyd minder reagearret, wol echt suf is. We krije ek muoilik, krije we him oan it iten en uh, no ja, ek wol dusdanig tam, of suf, dat er soms wat foar sich út staart, dat ik tocht, ik wol der toch even mei hinne.
Boartet er noch wol of sit er, sit er wêr't er sit?
No, soms boartet er wol, mar soms dan sjogge we ek dat er yniens uh, stoppet mei boartsjen of dat er even, der even net by is en dan dêrnei wol wer fierder giet, of.

As er in protte sliept ek.
Ja, hè? Hy sliept mear as oars?

Uh, no, we merke no wol dat er, hè, normaal dan sliept er middeis even en dan jûns wer, mar no hat er, no, miskien toch wol trije kear deis dat er echt wol in oere oan it sliepen is.

Dy ferheging, dy wie de hiele tiid uh, no, wat heger, mar no fan 'e moarn ha we de temperatuer opmetten en toen wie it achtentritich acht. Dat fine we, foaral mei sa'n lyts jonkje, toch wol spannend.
Ja. En je sizze fan hy hat al wol wat langer ferheging. Hoefolle dagen is dat al?
Dat is tink ik de twadde dei, de dei neidat we de plakjes foar it earst sjoen hienen, dat we foar it earst de temperatuer ek even opmetten ha en dat wie dan, no, krekt lichte ferheging, mar uh.
Ja. En dan is it al in dei as fjouwer, fiif? Kin ik dat sa?
Ja, trije, fjouwer, tink ik, soe ik sizze.

En hoefolle drinkt er?
Uh, ja, dat ferskilt ek, mar dat, no, dat is ek ien fan de redenen dat we hjir toch hinne gien binne, je merke wol, juster en ek hjoed eigentlik noch, dat er no, benei net drinke wol.

En helemaal net? Of in pear slokjes?
Hy hat justerjûn wol in pear slokjes hân, mar eigentlik tidens de dei ek net in soad en hjoed is it ek noch net slagge om echt wat binnen te krijen.

Nee, hy hat noch in luier om, ja.
En binne dy, binne de luiers wiet of is it?
Dat falt ek wol ta.
Dat se drûger binne as oars?
No ja, minder inderdaad, ja. Hè, soms dan sil ik him in skjinne luier jaan, mar dan hie it eigentlik net hoeven.

Ja. In oare kleur, kinst dat in bytsje sjen?
Miskien wat ljochter, mar.
Ja, ja, en de ûntlêsting?
Uh, dat is tink ik noch wol, no, like faak as oars. Mar inderdaad, watst seist, it rûkt al wat apart.

No, hy klaut der wol in soad oan, mar dat hie ik eigentlik ek wol ferwachte.

Ja, it is ferskriklik.

Nee, en ha jim der ek wat salve op dien of yts? Of?
Ja, dêr brûke we wol salve foar inderdaad.

Ik sjoch inderdaad dat de temperatuer achtentritich acht is. En uh, ik fyn him ek wol in bytsje, ja, hoe moat ik it sizze, wol in bytsje afwezig, in bytsje sloom.
Ja. Ja, dat fûnen we sels ek hear.

Dus ik sjoch even uh, dan meist wol even him helpe om even syn klean út te dwaan, allinnich de ûnderbroek mar even oan, en dan kin ik even sjen hoe't dy plakjes derút sjogge. Ja, ik fyn se ek net, net hiel frjemd út sjen ofsa.
Nee. Nee, mar we fûnen wol, hè, links yn 'e earmtakke dan, no, dêr sjocht it der it mâlst út.
Ja, ja, dy is ek wol wat fizich sjoch ik.

Mar goed, om dêr no sa siik fan te wurden. Uh, it is ferfelend, mar ik wol him toch in lyts prikje yn 'e finger jaan. Want dan kin ik even syn ontstekingswaarden mjitte, dus hy moat mar even by dy op skoat sitte en it docht even sear. Mar dan sjoch ik ek wol dat dy flink ferhege binne. dus ik tink uh, ik wol jo mar even nei de kinderarts stjoere. Want ik fyn him ek wat suf. Ik fyn him, hy hat hege koarts, toch wat drûge luiers. En dat ik dan tink fan ja, komt it dan fan dy wetterpokken? Ik wit it net, dus ik wol even, ik wol jim dêrhinne stjoere dat jim dêr hjoed ek, dêr straks ek noch even hinne gean.

Ja, want hy is mar lyts, hè, hy is noch mar trije. Hy hat al safolle dagen koarts en net drinke.

Of is dat muoilik te sizzen?

Mar uh, ik tink dat faak sil de kinderarts toch ek wat bloed ôfnimme, om te sjen wat der oan 'e hân is. En miskien seit er ek wol, dat er toch sa útdrûge is, dat er even oan it ynfús moat en wer even moat. Dat kin ek hear, want ik fyn him wol, ik fyn him dêr wol wat ferskynselen fan hawwen.

Ja, en normaliter is dat ek sa.

Mar ik fyn him wol uh, ik fyn wol dat se der even nei sjen moatte. En ja, dan, dan moat de kinderarts dêr even oer beslute.

Dus goed dat jim hjir kaam binne.
Ja, no, fijn om dat yn elts gefal te hearren.

Goed, dogge we dat.

Ja, yn elts gefal dankjewol.
Ik hear wol wer fan de spesjalist hoe't it, hoe't it komt.
Goed.